No, goeiemoarn.
Goeiemoarn.
Ja, ik, ik bin hjir want ik ha wat lêst fan klachten de lêste tiid. Uh, ja, it sit eigentlik in lyts bytsje sa. Uh, no, sa't jo sjen kinne, ik bin wat te swier en wy hawwe wat hertproblemen yn 'e famylje. En no't ik wat âlder wurd, ik bin no, no ja, in jier as, ik bin no trijenfjirtich. En no meitsje ik my hieltyd wat mear soargen oer dat ik miskien ek wol wat hertklachten ha. Sa't ik sei, it sit by ús yn 'e famylje, ús heit, dy hie, no ja, syn earste hertoanfal doe't er achtenfjirtich wie. Ik ha twa âldere sussen en dy hawwe beide in te heech golesterol en ha beide ek wat, wat hertproblemen. Uh, no ja, no bin ik eigentlik in lyts bytsje bang dat ik ek in te heech golesterolgehalte haw yn myn bloed. Uh, ja, en dêrom tocht ik, ik moat toch mar ris even in kear del. Om te sjen, ja, oft ik dêr lêst fan ha. Want ik ha fierder noch gjin hertklachten, foar safier't ik. Ik, ja, ik wol eigentlik ek foarkomme dat it gebeurt, want ik ha toen sjoen hoe't dat mei ús heit gie, en dat wie net in byld dat ik foar mysels ek woe yn 'e takomst. En ik ha wat oan 'e, oan myn rjochterpols, haw ik ek wat in fertsjokking. Uh, en dat wie eins foar my wol de direkte oanlieding om even del te kommen.
No, dat is allinnich mar fijn dat jo even lânskaam binne en uh, jo ha al hiel wat ferteld oer jo heit en oer jo susters. Uh, dy ferdikking yn jo pols, ja, dat hat net sasear te meitsjen mei, hè, eventueel in te heech golesterol of sayts. Uh, binne jo al te bloedprikken west? Want ik kin noch niks fine yn it dossier.
Nee, ik ha noch net te bloedprikken west.
Oké. No, dan liket my handich dat we dat ek yn elts gefal even ynsette. Uh, jo krije fan my in ferwizing, dy ûntfange jo yn 'e mail en dan kinne jo sels even nei it sikehûs gean om bloed te prikken.
Oh, dat dogge jo net?
Nee, dat dogge wy hjir net. Nee, nee, dat docht, dat dogge se yn it sikehûs. Uh, wy ha hjir de romte net foar. Uh, dy útslach, dy kinne we letter wolris even in kear telefoanysk beprate. Uh, jo sizze sels al fan ja, ik bin wat te swier. Uh, jo roke ek foars ha ik wol sjoen. Uh, we witte fan minsken dy't, ja, te dik binne en goed roke, dat dy, ja, in gruttere kâns ha op hert- en faatsykten, want dat is natuerlik it probleem dêr't jo tsjinoan rinne. Dat jo, ja, der binne ferskeidene faktoaren dy't dêroan meiwurkje. Uh, en dat binne yn ieder gefal al twa. Uh, ha jo, sorry, wat soene jo sizze?
Hoe, hoe beynfloedet it roken sis mar it hert en de ieren dan? Want je hearre altyd, roken is natuerlik in katalysator foar bygelyks longkanker of oare longsykten, mar hoe hat roken ynfloed op it hert?
Uh, roken beynfloedet de faten en alle faten yn jo liif. Dus as dat no it hert is, of de lytste faten yn jo fuotten, it kin wêze dat dy faten, ja, sis mar ferhurdzje.

En as dy faten ferhurdzje, dan is der in gruttere kâns dat der stikjes loslitte en dêrtroch, ja, dat dy stikjes sweven gean mei alle gefolgen van dien. Mochten jo dêrneist ek noch in heger golesterol hawwe, dan ha jo noch in ekstra faktor dy't dêr yn meispilet en uh, dat moatte we natuerlik foarkomme.
Ja, en it roken an sich hat dus net ynfloed op it golesterol? Of hoe moat ik dat sjen?
Nee, dy hat op sich net uh, ynfloed op it golesterol yn dy sin, dat it heger of leger makket. Jo meitsje sels it golesterol oan, uh, der is in lyts part wat ja, troch it iten binnenkomt. Mar it liif is sa ynsteld, dat dy soarget derfoar dat der altyd genôch golesterol is, want der is ek foar in hiele protte oare saken is golesterol nedich. It is in boustof foar bijvoorbeeld it opnimmen fan fitamine D. Uh, dus it part wat jo sels beynfloedzje kinne om jo itenspatroan oan te passen, dat is ferhâldingsgewiis frij lyts.

Uh, no, oer it algemien advisearje wy om sa ûnbewurke mooglik te iten. Hè, sa weinich mooglik verzadigde fetten binnen te krijen. Ik sis wolris fan ja, sa lang as jo net daagliks oan 'e frituer hingje, dan falt it wol wat ta. Uh, mar uh, neist it iten, is foaral ek dat bewegen hiel erch belangryk. Hè, golesterol is in fet. De balâns yn it golesterol, dat is it alderbelangrykste wat der is. Dus as jo uh, ja, mear bewege en net even in eintsje kuierje, of net even in hûn útlitte, mar even flink switte, dat de jas út moat of dat de rits los moat, uh, dan ferbrâne je ek net allinnich de kaloryen, mar op in gegeven momint ek je fet. En dat is it belangrykste om dêr earst stappen yn te setten.

Nee, in eintsje kuierje allinnich, dat is hearlik foar de holle en dat is hearlik foar de gewrichten, mar systemysk gebeurt der dan net safolle yn jo liif.
Oké, oké. Ja. Ja, ik ha ek wolris heard, der in soart, in goed en in min golesterol is? Dat hie ik lêzen, want ik hie, no ja, alfêst even Googele. Ja, kloppet dat? Wat is dêr dan it ferskil tusken?
Uh, ja, yn 'e volksmond wurdt der inderdaad sprutsen oer it slechte golesterol en dan ha se it oer it LDL. Uh, en it goede golesterol. No ja, sa swart wyt is it net, it is de balâns dêryn. Jo moatte it in bytsje sa sjen, it LDL kin sis mar hingjen bliuwe yn jo aderen. It HDL, lis ik wolris út, is de stofsûger. Dy hellet it derwei, dy bringt it wer werom nei jo lever en dan binne jo it kwyt. Dus as jo in hiel leech HDL hawwe, ja, dan docht dy stofsûger it net goed en dan, ja, bliuwt der mear hingjen.

No is it net sa, dat as jo wol verzadigde fetten ite, dat jo sizze fan no ja, ik yt allinnich it HDL, want sa wurket dat jammer genôch net. Hè, jo krije wol alles binnen.

Uh, mar dy balâns dêryn, is it belangrykste. Ik ha sjoen, dat jo hawwe gjin hert- en faatsykten yn 'e foarskiednis, dat is allinnich mar goed, hè, want dêrtroch uh, kinne we wat minder strang wêze yn wat de boppegrins is fan dat HDL en dy totale balâns.
Us heit hie it dus wol.

Ja. Ja, dus eigentlik, ien fan de earste stappen dy't jo sizze dy't ik nimme moat, is ik moat ophâlde fan roken en ik moat mear yn beweging komme. Mar ja, ik rook al fiventweintich jier en dat, dat is wol dreech. Ik doch alle jierren mei mei stoptober, dan hâld ik it twa dagen fol en dan sit ik wer oan in peuk. Ja, wat, hoe pakke je soks oan? Want dat is net maklik, dat is in yngripende feroaring.
Dat is seker in yngripende feroaring en wat we witte, is dat it, foaral it gedrach moat feroare wurde. Hè, dus it is net sa sear dat jo de nikotine kontinu nedich hawwe, hè, dat is mar in lyts part. Mar it gedrach, dus de mominten wêrop't jo sin ha yn in sigaret, uh, ja, dy moatte we ferfange. Hè, dus der binne wol coaches dêr't ik jo ferwize kin, dy't tegearre mei jo in plan opsette kinne fan hé, hoe gean we dit oanpakken? En dat is net sa dat dygene seit fan oké, blurren, dan en dan hâldst op, mar uh, dat is echt sa fan no ja, wat past by dy? Dy? hè, giest earst minderjen, krijst pleisters of nikotinekaugom? en dêrneist ek sjen fan ja, mar ja, der binne bepaalde mominten datst wierskynlik hiel erch sin hast yn in sigaret. Hè, moarns nei it wekker wurden of jûns nei it iten. Uh, dat binne de mominten wêr'tst dyn gedrach foaral feroarje moatst. En al dy mominten datst, ja, út gewoante in sigaret opstekst, dy binne frij maklik te feroarjen. Allinnich it is foaral saak dat it, uh, datst ja, dat gedrach feroaret wat by dy past.
Ja. Ja, presys. En jo ferwize my dan troch nei in coach dus.
Ja, dat is in mooglikheid, ja, ja.
Ja, en jo seinen, de ympakt dy't dit ha kin troch it ytpatroan te ferminderjen, dy is mar beheind. Uh, ja, wat kin ik dan fierder wol echt dwaan noch om it omleech te krijen?
No ja, it is dus earst even de fraach fan hoe heech is it?

Uh, hè, en oan 'e hân dêrfan, sjoch, jo binne hûndertfiventritich kilo, jo binne in goede ien fiventachtich, hè, dus dat betsjut wol dat jo hast fjirtich kilo te swier binne. Hè, en dat allinnich al soarget derfoar dat je in gruttere kâns hawwe op hert- en faatsykten. Ik sjoch bygelyks ek, jo hawwe bêst in grutte búk. Uh, dy búk is noch wichtiger dan it gewicht. Dus it is echt saak om dat gewicht nei beneden ta te krijen, want dat is net allinnich belangryk om hert- en faatsykten te foarkommen, mar bygelyks ek om sûkersykte te foarkommen yn 'e takomst. En dêr ha jo net op dit stuit lêst fan, dat sizze jo ek, en dat sil folgjende moanne ek net sa wêze, mar as jo foarby de fyftich binne of rjochting de sechstich, dan kin it bêst wêze dat jo liif steeds mear muoite krijt om ûnder oaren ek dy bloedsûkers ûnder kontrôle te hâlden.

Uh, de búk bestiet, bestiet út, ja, fet. Uh, dat fet moat opromme wurde. Uh, en dat liif, dat, it opromjen dêrfan, uh, ja, dêr ûntstean ontstekingswaarden. Uh, dus jo binne feitlik yn in konstante staat fan in ontsteking. Net hiel bot, net sa as by in longûntstekking of dat soart saken, mar wol, it slumert steeds. En dat soarget derfoar dat dat liif foaral beuzich is mei dat stikje, en net mei oare saken yn it liif, dy't feitlik folle belangriker binne.
Ja, oké.

En dat is dus in oar ferhaal dan dat je, je kinne wol mei hûndert kilo in flinke búk hawwe, en dat is dan gefaarliker.
Oké. No, dat is wol goed om te witten. Dat wist ik allegear net. Uh, no ja, en is it te hege golesterolgehalte, is soks erflik?
Yn sommige gefallen is dat erflik.

Uh, ik ha echter noch noait sjoen, sa lang as ik dit wurk doch, dat ik ien troffen ha dat it sa is. Minsken sizze wolris, fan ja, myn sus, inderdaad, dy hat it, dus ik haw it ek. Uh, mar by in erflike foarm, uh, wy hawwe it dan oer familiêre hypercholesterolemie, uh, is it sa dat, uh, dat golesterol echt hiel heech is, en dan ha ik it oer wearden boppe de sân, acht, mar ek hast net te beynfloedzjen binne troch beweging en iten. Uh, en ek de normale medisinen dy't wy dêrfoar jouwe, dat dat niks docht.
Dat is frij seldsum.
Dat is frij seldsum, ja. Mocht ik yn 'e gaten krije dat dat it gefal is, dan stjoer ik jo troch nei it sikehûs, uh, wêr't se dus mear ûndersyk dwaan kinne dêrnei.
Oké. Oké, dat is goed. Uh, ja, jo seinen, sân, acht is in hege wearde. Wat is it, wat moat it wêze eins? Wat is normaal?
Foar jo leeftiid soe it it bêste wêze as it ûnder de twa komme njoggen is, ja.

En dan is it heus net sa dat as it trije is, of krekt boven de trije, dat dat risiko yn ien kear in hiel ein heger wurdt. Uh, mar it is wol sa dat nei mate we âlder wurde, uh, wurdt dy oanmaak fan golesterol ek oars, dus dan sil hy yn 'e rin fan 'e jierren ek oprinne.
Ja. Presys, oké. En dat kinne se dus fêststelle mei in, mei in bloedûndersyk sis mar, mei it bloedprikken.
Ja, kloppet, ja.
Oké, dus dat is de earste stap dy't we no ûndernimme moatte.

En stel, no ja, der komt út dat it echt te heech is, mar ik begjin mei ôffallen en ik hâld op fan roken en no, ik meitsje yngripende feroaringen yn myn libbensstyl, en it golesterol giet net omleech, wat moatte we dan dwaan?
As it golesterol dusdanig heech is en alles wat jo dien hawwe, dat is net genôch, dan kinne we medisinen ynsette.

Dat kin, ja.
En wat dogge dy medisinen?
Dy medisinen, dy soarget derfoar datsto minder golesterol oanmakkest.
En, mar binne dat gefaarlike medisinen, of?
No ja, medisinen hawwe natuerlik altyd syn bywurkingen en dat betsjut net dat jo dat ek krije, mar dat, dat hâlde we ek yn 'e gaten, hè, meastentiids is it sa, nei de start fan dy medisinen, hawwe we nei fjirtjin dagen even telefoanysk kontakt, sa fan hé, hoe giet it? Hast klachten? Uh, eventueel kin ik fjirtjin dagen letter nochris in kear belje, as it allegear goed is, dan meitsje wy nei in oantal wiken in nije ôfspraak om te sjen uh, hè, dan gean jo wer te bloedprikken om te sjen fan ja, wat ha dy medisinen no dien? Dat golesterol, dat kletteret net metien nei beneden. It is net sa dat as jo moarn in medisyn nimme en dat dy fuort nei beneden giet, dat hat echt wol in pear moanne nedich om uh, om ja, sjen te litten wat dy kin.

De measte bywurking dy't ik hear, dat hat toch te meitsjen mei spierpine. Hè, uh, statine is in medisyn dy't de, ja, stoffen, enzymen út je spieren pakt en úteinlik brûkt dy mear dan dat jo oanmeitsje kinne, en dêrtroch kinne jo spierpine krije.

Uh, dat kin gebeure, dat jo mear spierpine krije bijvoorbeeld nei it sporten, of nei it rinnen, mar it kin ek wêze dat jo moarns wat strammer fan bêd ôf komme.

Ja. Mar dat is te oersjen, as it ek echt fertuten docht. Uh, ja, as ik it golesterol omleech krij, dan soarget dat der dan ek foar dat ik in minder grutte kâns ha op, no, in hertynfarkt of oare echt serieuze hertkwalen?
Dat stikje wol. Der is natuerlik net allinnich it golesterol wat dêr wat, hè, wat dêr op ynfloed fan hat. Uh, mar yn dat stikje, dat ha jo dan yn prinsipe wol yn balâns en dy kâns is minder grut, ja.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

Ja, dat liket my in goed idee. Ik wol graach noch wol even wat ûndersiken dwaan. Uh, ik gean jo bloeddruk even mjitten. Uh, jo meie jo linkerearm even ûntbleatsje. Ik mjit jo bloeddruk even twa kear achter mekoar. Earste kear moat ik him even opsykje, dat klinkt altyd hiel erch raar, mar dan wit ik ûngefear wêr't er sit. en de twadde kear, dan kontrolearje ik dat noch even. Uh, dan ha we ek even in soart fan startwearde. No gean ik derfan út dat, hè, wy kenne elkoar net sa goed. Jo fine it miskien allegear wol in lyts bytsje spannend, dus hy kin bêst no wat heger wêze. Dat hinderet niks. dat is frij normaal. Uh, ik gean ek even jo hertslach mjitten. Ik ha hjir in apparaatsje. Ik sis wolris, dat is foar luie susters. Froeger moasten we telle op in horloazje, mar no sko ik wat om jo finger en dat apparaat lit sjen fan no ja, hoe regelmatich tikket jo hert en hoe snel giet er dan? Uh, tegearre mei de bloeddruk en wat ik hear troch myn stetoskoop, uh, hear ik ek oft der ûnregelmjittichheden yn sitte, ja ofte nee.
Oké. No, dan dogge we dat earst. Hoe binne de wearden?
Dat liket hartstikke bêst. Jo bloeddruk is hartstikke moai, hûnderttweintich om tachtich en jo hert.

Dat is hiel normaal foar jo leeftiid. Uh, de hertslach is trijentachtich, uh, dy giet moai stadich, tikket moai troch, dus dat is fierders prima.

Nee, op dit momint gjin reden foar soargen dêr.

Nee, absolút net.
No, dat is moai. Uh, moatte jo oars noch dingen ûndersykje?

Uh, by mannen is it sa, dat de búkomfang net grutter wêze mei dan ien meter twa. As dy grutter dan dat is, dat suggerearret dat der toch, ja, mear fet yn 'e búk sit dan wat we graach wolle. Uh, dêr stiet de weechskaal. Jo meie dêr wol even op stean gean.
Oei, hûndertfjirtich, dat is noch mear as dat ik tocht.
Ja, mar ja, dat is, dat kin, hè, dit is in hiel âlde, in hiel âlde weechskaal, mar wol ien dy't altyd goed ijkt is. Uh, dit is foar my myn útgongspunt, hè, dus dit skriuw ik ek op. Uh, no pak ik even myn mjitlint. Jo meie wol even jo trui omheech dwaan, dan sil ik even it mjitlint deromhinne dwaan. Uh, jo búk is ien sechstjin. Dus dat betsjut dat de búk wol wat grutter is dan wat we graach wolle.
Fjirtjin sintimeter.
Fjirtjin, ja, en dan sitte jo ek noch oan de maks, hè, dus we ha him natuerlik leaver leger. Ek dizze wearde gean ik opskriuwen en uh, as jo uh, toch jo leefstyl wat feroarjen gean, gean wy oer in oantal moannen ek sjen kinne fan hé, is dêr wat gebeurd mei dy búk?

Dat sil net snel gean. Hè, dat is net sa dat jo binnen no time fiif sintimeter smeller wurde. Uh, mar it giet derom dat it net mear wurdt en dat der sa no en dan wat ôf giet, dat is al winst.
Oké. As ik it wol echt struktureel nei hûnderttwa krije wol, hoe lang moat ik dêr, ja, oan watfoar tiid moat ik dan tinke, dat dat duorje kin?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
Uh, jo kinne sels oan 'e slach gean, jo kinne, hè, sels nei de sportskoalle gean of in oare aktiviteit útsykje, wêrtroch't jo mear yn beweging komme. Ik kin jo ek ferwize nei in, uh, dat neame wy in GLI-trajekt. Dat is foar minsken mei in BMI boven de fiventritich. Uh, dat betsjut dat jo lingte en jo gewicht, ja, jo kinne ek hast sizze, jo binne te koart foar jo gewicht, hè, uh, mar, dat dat net goed is. Uh, dat is in gecombineerde leefstijl interventie en dat betsjut dat jo twa jier ûnder begelieding jo leefstyl feroarjen gean, wêrby't de earste seis moanne sear yntinsyf wêze sil. Uh, dat is net frijbliuwend. Uh. Uh, mar jo krije wol uh, sawol begelieding fan in fysioterapeut, as fan in diëtiste. Dus op beide flakken wurde jo begelied om uh, jo leefstyl te feroarjen.

Uh, dat soe, dat is noch in mooglikheid, of datsto seist fan no ja, ik wol dat toch earst sels besykje, want it past my net, ik ha it drok mei it wurk, uh.
Ja, want jo sizze, it is in yntinsyf trajekt, mar moat ik der dan oan tinke dat ik alle dagen trije kear by in spesjalist sit, of hoe sjocht dat, soks derút?
Nee, it is yntinsyf it earste healjier. Yntinsyf yn 'e sin fan, ja, jo geane nei in fysioterapeut, dy giet ek mjittingen dwaan, dy mjittingen hawwe ek te meitsjen mei hoefolle kracht ha jo, hoe is jo kondysje. Dêrneist komme jo by in diëtist, dy't jo fiedingspatroan yn kaart bringe sil. Uh, mar ek wurdt der fan jo ferlange dat jo nei byienkomsten gean en dat sil yn groepen wêze, oer, ja, dat kin hiel breed wêze, dat kin oer de mate fan beweging wêze, mar it kin ek oer sliep gean. It kin ek oer, by froulju bijvoorbeeld, oer de oergong gean. It kin, hè, dus der binne ferskillende ûnderwerpen dy't oanbean wurde en wêr't jo sels fan sizze, ja, dêr ha ik wol, dêr ha ik wol ynteresse yn. Hè, want ja, yn welke manier docht sliep wat mei myn gewicht? Hè, uh, dus dat sil ik tink ûngefear ien kear yn 'e moanne wêze. Tuskentroch ha jo noch wol fia zoom bijvoorbeeld noch wol kontakt mei de diëtist foar fragen, foar dingen wêr't jo tsjinoan rinne. uh, dat soart saken. Nei in healjier wurde jo wat mear loslitten, hè, want we witte dat hiel faak kinne we bêst wol dingen feroarje. Feroarje en dat hâlde we ek wol fol. Fol, allinnich it wurd folhâlden seit al fan ja, ik fyn dit net hiel erch leuk, hè, uh, en it giet der natuerlik om dat jo dat dwaan bliuwe. Dus nei in healjier wurde jo wat loslitten en dan uh, kin it sa wêze dat jim, no ja, ien kear yn 'e, ik neam mar wat, seis of acht wiken ek kontakt hawwe om te hearren fan hé, hoe giet it no? It no? uh, hast noch fragen? Binne der dingen dêr'tst tsjinoan rinst, watst hiel ferfelend fynst? Dat jo it op dy manier wat bystjoere kinne. Do bist degene dy't it dwaan moat, en do moatst oanjaan watst nedich hast.
Ja. Ja, dat is wol, klinkt wol frij yntinsyf inderdaad. Want ik sliep ek wat minder de lêste tiid, mar dat kin dus ek te krijen hawwe mei oergewicht?
Kloppet, ja. We witte, dat as minsken oergewicht hawwe, dat dy bijvoorbeeld sneller snurke. En as je snurke, dan is jo, ja, komme jo net yn in djip genôge sliep. Wy gean yn 'e nacht, gean wy troch ferskillende sliepfazes hinne. En dat giet, hè, dat binne der fjouwer. en we gean heus net fan ien nei fjouwer en wer werom. Werom, mar we witte wol dat je bepaalde fazes ha moatte sadat dat liif sis mar reset wurdt. Dat dat liif echt tot rêst komt. Uh, we witte fan snurken bijvoorbeeld of fan ademstops, dat dy der, it ferhinderje dat dat gebeurt. Gebeurt en dat kin, dat hat mei oergewicht te meitsjen mar dat hat ek te meitsjen dat je bijvoorbeeld dêrtroch in hegere bloeddruk krije kinne.
Oké. Ja. Ja, want ja, ik snurk ek bot. Myn partner, dy leit al op in oare keamer, want dy kin it net mear oan. Dy leit de hiele nacht wekker altyd. Uh, dus ja, dat is wol ferfelend.
Ja. Ik tink dat we even ien ding tagelyk dwaan moatte, hè, want oars witte we ek net oan welk knopke we draaie moatte en wat it effekt dêrfan is.
Net alles kin tagelyk.

Dat net, oké. Nee. Uh, no ja, dat is op sich wol, wol fijn. Uh, snurken hat faak te meitsjen mei in net goede trochgong fan de noas. Hè, dus dat is likegoed hiel erch ferfelend, mar hat in oare oarsaak. Uh, wy soenen op den duer nochris in kear in sliepûndersyk dwaan kinne.

Hè.

Wurde jo moarns ek hiel erch wurch wekker? Dat je tinke, potver.

Alle dagen, ja.
En sliepe jo oerdei dan ek noch wolris even?
No, in pear hazzesliepkes, lyts, lyts knipperke tusken de middei, nei it iten, mar ja, oars net, want sjoch, ik bin ek de hiele, hiele dei oan it wurk. Dus je kinne ek net sizze, oh, ik bin alle dagen tusken ien en twa even in oere op bêd ofsa. Dat, dat kin net. Uh, no, ik wurkje as strjitlizzer, dus in soad bûten. Ja, ja, no, op strjitte gean je ek net.
Nee, nee, dêr kinst net lizzen gean, nee. Nee, nee, dat fine dyn kollega's fêst ek net goed, nee.

En de baas ek net, nee, seker net. Uh, wurdst der nachts ek wolris wekker fan, fan it snurken sels?
Uh, nee sels net.

Ik wurd der net wekker fan.
Nee. Uh, as jo moarns dochs wol wurch wekker wurde, dat betekent wol datst net in kwalitatyf goede sliep hast. Uh, we kinne bêst, we ha, sommigen ha bêst genôch oan fiif of seis oerkes sliep yn 'e nacht. Uh, en dy sliep is kwalitatyf hiel erch goed. Hè, dus dan giest hiel maklik dy fazes troch en komt dyn liif tot rêst. Uh, troch it snurken, ja, komsto blykber uh, dêr net oan ta en kinsto wol njoggen oeren op bêd lizze en noch tinke fan potverdorie, ik koe de maraton fannacht wol draafd ha. Sa. It is wol in ding wêr't we wol even nei sjen moatte.
Ja, want kwaliteit fan sliepen is dus better as kwantiteit sizze jo.

Fiif oeren goede sliep is better as njoggen oeren minne.
Ja, absolút. Ja, ja.
Oké, ja, dat wist ik ek net. Ja, ik ha foaral yn 'e, ja, it wurdt no wat hjerstich, yn 'e hjerst en yn 'e maitiid ha ik der it measte lêst fan, want ik ha ek heakoarts, dus dan giet myn noas altyd hielendal tichtsitten. Ja, dan lis ik, dan wurd ik altyd, altyd wurch wekker moarns.
Ja. Ha jo ek noasspray ofsa dêrfoar? Wat je.
Ja, mar dy, as it hiel slim is, echt, no ja, yn 'e iere maitiidsmoannen, dan, dan hellet it net altyd likefolle út.
Nee. En binne jo, ha jo dêr ek wolris ûndersyk nei hân? Fan wêr't it dan oan lizze kin dat jo dêr sa, wêr't jo op reagearje?
Nee, ha ik eigentlik noait dien, want ik tocht ja, it is eigentlik altyd sa west, ik ha it al sûnt dat ik lyts wie. Uh, no, ik bin no trijenfjirtich, dus ik ha eins in soart fan akseptearre dat it sa is.
Ja. Ja, dat begryp ik, dat dat sa giet, allinnich ûndertusken binne je inderdaad wol âlder west, uh, wurden, gelokkich. En dan kin in minne sliep likegoed in faktor wêze om klachten te krijen fan it hert of fan 'e faten.

Hè, wat ik krekt ek al sei, hè, mei hege bloeddruk, dat wurket it wol yn 'e hân.

Uh, dus ik tink dat dat wol saken binne wêr't we even nei sjen moatte. Uh, ik wol ek graach witte welk medisyn oft jo dêr no foar brûke en spesifyk hoe faak. Uh, om te sjen fan ja, is dat dan afdoende, of moatte we gewoan noch wat oars ynsette? Om dat, no ja, toch foar elkoar te krijen.
Ja, ja, presys. Ja. En in slieppiltsje, is soks in oplossing? Of sizze jo no, dat moatte we mar net dwaan?
Nee, dat gean we net dwaan. Nee, slieptabletsjes, dan kinne je miskien wol makliker ynsliepe, mar dat docht net safolle mei de kwaliteit en uh, it is natuerlik belangryk om de oarsaak te finen, uh, yn pleats fan derfoar te soargjen dat we jo gau yn sliep krije, want dat jout niks. Nee, en boppedat, jo binne strjitlizzer, hè, jo binne in protte op paad. Uh, fan slieptabletsjes witte we ek dat it gewoan hiel gau, ja, je kinne wat duf yn 'e holle wurde.

Gean jo altyd wol op 'e selde tiid nei bêd?
Ja, faak wol. Ja, yn it wykein wolris wat letter fansels, want as je in jûn yn it kafee sitte, dan wol it noch wolris nachtwurk wurde, mar troch de wyks lis ik eigentlik altyd wol om alve oere op bêd.
Ja, en sjogge jo dan ek noch telefyzje of sitte jo lang op jo telefoan?
Ja, ik sit jûns wol faak oan in skerm. Mar ik besykje wol om dat te ferminderjen, mar ja, it is sa maklik, hè.
En op welke manier besykje jo dat dan? Om it te ferminderjen.
No ja, troch bygelyks it lêste healoere foardat ik op bêd gean net mear de skermen derby te hawwen. Mar ja, je binne noch wol wekker en je moatte wol even wat te dwaan hawwe, dus dan ferfele je je gau en dan pakke je toch wer gau de telefoan derby.
No ja, hè, it skermljocht, dat hat op sich hat dat niks mei it snurken te meitsjen, mar jo wurde wol steeds prikkele. En der is op sich niks mis mei om je te ferfelen, hè, as jo eventsjes wekker lizze, dat is prima, hè, dat hinderet niks. Mar as jo kontinu, ja, josels mar prikkels jouwe om yts te sjen of te lêzen of wat dan ek mar, uh, dan sil dat momint fan ynsliepen mar foaral it rêstich ek ynsliepen, sil fertrage reitsje. En leart jo liif ek fan ja, ik lis wol op bêd, mar ik hoech skynber net te sliepen.
Mar lêzen is dus ek net goed foar it sliepen.
Lêze is prima, mar út in boek.

Hè, dus it is foaral it ljocht fan in telefyzje of fan in telefoan dy't ús harsens te, te lang dwaande hâldt. Uh, wêrtroch't, ja, dy sliep úteinlik útsteld wurdt.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

No ja, it is, je moatte natuerlik altyd dwaan wat by dy past. Hè, ik sis net datst lêze moatst, ik sis allinnich fan ja, it is net handich om totdat je je eagen ticht dogge dy telefoan beet te hawwen. Hè, jo kinne gerêst even gewoan rêstich lizze, uh.
Ja, want sjoch, ik tink, dat hat ek ynfloed op it sporten bygelyks, want dan sliepe je bin, en binne je dêrnei, no ja, dan gean ik om alve oere gean ik op bêd, sân oere bin ik derôf, healwei achten bin ik oan it wurk, dan bist de hiele dei oan it strjitlizzen. No, dat is in swier berop, no, foar it liif. No ja, dan komst thús en dan hast jûnsiten hân en dan bist út 'e liken, ja, dan gean je net mear nei de sportskoalle of noch te draven of te fytsen of wit ik it wat. Want no ja, goed, dêr ha je gewoan de enerzjy net mear foar. Dus miskien is it ek wol in tûke set om it sliepen wat oan te pakken, want dan ha je foar de rêst ek mear enerzjy.
Ja, no, dat is, dat is absolút it probearjen wurdich. Uh, feroarje net alles yn ien kear. Hè, want dat is ek sokyts, dat wurket faak net. Besykje earst mar ris dy telefoan earder, hè, fuort te lizzen en uh, sjen wat dat docht.
Oké, ja, dat is miskien wol in goede. Ja, no, dan ha we al in hiele rits oan maatregelen dy't ik nimme kin yn myn libben. Uh.
Ha jo noch fragen oer it ien en oar?
No, ik moat it eigentlik allegear even wat, wat delkomme litte, want it is in soad natuerlik. No, it giet wol om it feroarjen fan de hiele libbensstyl. No, en dan it is ek net even eat dat je fan de iene op de oare dei dogge, dus je moatte wol even.
Nee, en dat moat ek absolút net. Hè, dat is net, dat wurket ek net. Hè, dus sjoch even wat foar jo op dit stuit maklik te feroarjen is en lit de rêst even.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
Ja, dy mail ik jo daliks, uh, en ik tink dat it goed is dat ik dan oer fjirtjin dagen even in herinnering yn myn aginda set en dat ik jo even dêroer belje.
Oké, jo nimme dan it kontakt op, ik hoech net inisjatyf te nimmen.
Nee hear, ik nim even kontakt op. Binne jo altyd wol berikber, of sizze jo fan no, bepaalde tiden absolút net?

Oké, no, ik belje. Mochten jo net opnimme, dan sprek ik even wat yn en dan besykje ik it letter noch eventsjes in kear.